As jim der klear foar binne, kinne we los.
Ik bin wol klear ja.
Ik ek. No, goeiemiddei. Ik bin Johanna, ik bin de kwaliteitsferpleechkundige hjir yn it fersoargingstehûs. Jo wenje hjir no al in koarte twa moannen, hie ik, út 'e holle.

Mar ik tocht, no we hawwe mekoar noch noait sjoen.
No ik ha it hjir net nei de sin hear.
Jo hawwe it hjir net nei it sin.
Nee ik ha echt
Nee. Dat is dúdlik. Fertel.
No, ja, ik mei niks, ik moat alles, en ik wol niks. Dus ik fyn der gewoan niks oan.

Ik fyn der gewoan helemaal niks oan. Nee.

At it oan my lei dan pak ik de hiele rotsoai hjir yn en dan, dan gean ik nei hûs.
Want wêr komme jo ek alwer wei?

Snits. Ja. No, dêr wenje je, dêr hawwe jo wol moai wenne.

Ja, fertel my wat. Dêr, prachtich oan it wetter, ik hie alles. En, mar myn bern ha sein fan, it kin net langer. No ik sei, it kin wol langer. Mar ja. En no sit ik hjir.
Dy striid hawwe je dan dus ferlern ha ik begrepen. Ja.
Ja, dy ha ik ferlern.
Mar yn Snits, oan it wetter, koene jo de Alvestêdetocht dan ek meisjen?

Ja, fanôf, fanôf, ik wenje der no, ik wenne der al hiel betiid. Fanôf de earste Elfstedentocht, al fanôf njoggentjintrijensechstich. Ik ha se allegear besjoen.
En ek meiriden?
Ik ha, nee, nee, dat giet wat raar no.
Dat giet wat te fier. Dat giet wat te raar. Ja. Mar wol allegear meisjoen.
Allegear meisjoen. Allegear foarbykommen sjoen. Ja, en no sitte je hjirre hè. No kinne je niks. Je moatte alles. Je wolle. Je wolle ek niks.
Nee, jo wolle ek niks. Jo wolle echt, jo wolle de hiele dei yn bêd sitte.
Ja, ja. Myn frou is ferstoarn, myn bern dy wenje fier fuort. Omkes en tantes en alles, ik bin eigentlik allinnich hjir.

Dus uh. Om myn part hoecht it net mear.
It is wol klear. It is wol leuk west.

As it sa moat hoecht it net mear. Dus ik begryp dat jo eigentlik de hiele dei gewoan in bytsje yn bêd lizze wolle en helemaal niks. Jo wolle helemaal niks.
No dêr komt it eigentlik wol op del, ja. Ik wol ek net mei ien wat te dwaan. Nee.

Nee, jo kinne prate wat jo wolle, mar.
It hoecht, it hat allegear gjin sin mear.
Nee it hat totaal gjin sin mear. Nee.
Nee. Nee. Wat, hienen jo froeger ek hobbys?
Ja, ik mei graach fiskje.

No nee, dat net, nee gewoan lekker sels fiskje. Ik hie bêst wol in drokke baan en dan gie ik saterdeitemoarn of sneintemoarn gie ik lekker even te fiskjen. En dan siet ik lekker oan 'e kant, en dan kamen de bern ris even del, en dan, no, dat wie moai fiskjen. Bakje kofje derby, ja fantastysk. Echt super. Ja. En dat kin hjir ek net hè. Je hawwe hjir ek wol in fiver hjirre, mar ja ik wit net oft dêr wol fisk yn sit en ik ha hjir, en ik ha ek gjin angel dus uh.
Nee. Nee. Mar hawwe jo it ek alris frege oan ien oft dat koe?
Nee, dat ha ik net dien. Nee. Want it sil toch wol net kinne.

Jo tochten, de bern litte jo hjir achter en súkses? Ja.
Ja, heit ret sich wol. En wy ferkeapje it hûs wol. Hup, huppetee. Ja. Want sa giet it meastal no? Ja.

No sa kaam it op my wol oer. Ja.
Mar goed. Oan de oare kant jo waarden út jo hûs helle en ik net, dus miskien ha ik ek minder rjocht fan sprekken.
Nee want dat is echt, dat is net moai hear.
Nee, nee. Mar wêrom gie it thús net mear dan? Folgens de bern?
No se seiden dat ik in bytsje verward rekke en sa, en ik koe ek net mear foar mysels soargje. En ja, ik paste net goed mear op mysels, mar ik die alles noch hear. Ja. Ik waske my, ik siede iten, en ik die echt alles noch. Ja. Ja. En dat gie folgens my ek wol goed.

Mar ja folgens de bern dus net. Nee.
Nee dy bern ek altyd. Ja. Mar goed, even werom op, no ja jo sitte no hjirre, der hoecht niks, ik hoech ek neat te probearjen, mar ik wit tafallich al dat we hjir, we hawwe hjir wol frijwilligers omstrunen en dy wol mei jo.
No dy ha ik noch net sjoen.
Nee. Mar jo komme ek net de keamer út.
Nee omdat ik der gewoan niks oan fyn.
Nee. Nee. Mar ik wit wol dat hjir frijwilligers binne dy't mei jo echt wol even te fiskjen wolle.
Oh. Oh. No dat, ik bin benijd.

Nee mar dat die ik froeger ek altyd hear, nee.
Oh, dat diene jo ek net, nee.
Nee ik siet gewoan lekker te fiskjen. En at it dobberke dan ûnder gie, dan.
Ja. Mar ik wit ek wol dat der, der binne ek wol frijwilligers en dy wolle dat heus wol even mei jo dwaan. Der is hjir sels in âld-wedstriidfisker dy't frijwilliger is. Ja hear, dy wol echt wol mei jo te fiskjen.
Oh, miskien, ja dat sis ik, ik ha noch gjin frijwilliger sjoen, mar.
Nee, nee.

Nee. Mar ik sjoch jo eigentlik net sa faak op 'e gong. Ik sjoch jo hjir net echt omstrunen.
Nee, it binne allegear âlde minsken hjirre, dus. Dêr hoech ik net om te strunen.
Nee, nee, nee. Mar stel, want ik wit bijvoorbeeld moarns hawwe se ek wol in kofjemomint. Mei in gebakje. Yn 'e grutte wenkeamer.
Oh, in gebakje. Dat komt, altyd wol lekker.
Ja dat tocht ik.
Ik wol graach in stikje gebak.

Oh, miskien, no ja dêr wit ik hielendal niks fan.

Mar dêr sille jo ek noait wat fanôf witte at jo op dy keamer bliuwe.
Nee dat is ek wol wer sa natuerlik.
Ja. No snap ik wol, it is fansels, ik kin my net foarstelle hoe't it is om plots myn hûs út te moatten at ik it sels net nedich fyn. En myn moaie plakje dêr yn Snits achter te litten.
It is ferskriklik.

Mar, hè, jo binne hiel negatyf, wat ik snap, mar it is net sa dat hjir helemaal niks is. Der binne noch bêst wol in soad dingen wêr't jo even mei meidwaan kinne. It fiskjen bijvoorbeeld, hè der binne hjir wol frijwilligers dy't jo even helpe wolle. No, it kofjedrinken yn 'e wenkeamer of de buorrel yn it Grand Café. Se hawwe hjir in dagbesteding beneden, dat klinkt wat lytsbernich mar dat is.
No mar dat hoecht om myn part net hear, nee. Dagbesteding dat fyn ik wol prima.
Dat fine jo prima.

Hâlde jo ek fan sjoelen?
Sjoelen. Sjoelen, ja froeger wol in protte sjoeld. Hè, mei de bern. Foaral op Sinteklaasjûn dienen we dat hiel faak.
Ja, ja. En klaverjasse?
Klaverjasse ek, ja. Ja, dat, ik siet altyd by in ferieniging en ien kear yn de moanne waard der dan klaverjast. Ja, dat fûn ik altyd wol hartstikke moai.
Ja. Elke tongersdeitemiddei yn 'e dagbesteding hawwe se klaverjastoernoai.
Okee. Okee.
Ja, jo kinne meidwaan. Mar ja, jo sizze ik wol niks.
Nee, nee, nee. No ja, ik sil deroer neitinke.
Ik sil deroer neitinke. En wat no, at ik even oan de ferpleechkundige freegje dêr by jo op de fleugel oft se dat miskien op 'e kalinder skriuwe. Jo hoege der niks mei te dwaan, mar dan witte je yn ieder gefal dat it der is.

Prima. Nee dat is hiel dúdlik. En fierders, no ja jo hawwe it ek goed bern, dy komme ek net sa faak del?
Ik sjoch se noait.
Nee. Nee. Nee.

Wêr wenje de bern?
Ja de iene wennet folgens my yn uh. Wit ik sa net. Bin ik ferjitten.
Nee, nee. Ja. Goed dat kin gebeure. Nederlân is ek sa grut.

In tablet? Nee dêr kin ik niks mei wurde.

Nee dat hoecht om myn part net hear.
Mar wat no at ik jo fertel dat jo mei fideobeljen op sa'n tablet dat jo de bern dan sjen kinne en de bern jo.

Jawol hear, ja seker. We hawwe wol in, no ja dat hjit dan in ynnovaasjeferpleechkundige, hoege jo fierder niks mei te dwaan mar dy is faaks wol wat mear spesjalisearre yn it oanlearen fan dat soart trúkjes by minsken dy't al wat âlder binne.
Oh ja, ja. Trúkjes, hè? Trúkjes. Ja, dy trúkjes ken ik wol.
Dy trúkjes kenne jo wol. No ja, stel sa'n ferpleechkundige komt even del mei sa'n tablet, it is allegear net sa muoilik, je hawwe der in pear knoppen op, sa'n tablet en ientsje derfan is fan sa'n grutte fideokamera. En dêr stean dan de kontakten fan de bern op, jo drukke derop en sy kinne gewoan fia de mobyl mei jo belje en je sjogge mekoars gesicht.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

Okee. Ja dat sizze se altiten hè.
Ja, dat sizze se altiten.

Nee. Mar stel.
Mar my hjir wol hinne bringe.
Ja. Dêr hawwe se wol tiid foar.
Ja, dêr hienen se wol tiid foar.

Ja, dêrom, dêrom. Dus dan hawwe we al besprutsen dat jo en dus hjir wol fiskje kinne, dat der ek wol spultsjes binne wêr't jo oan meidwaan kinne of kofjedrinke, dêr mei in gebakje of even in bitterbal op de freeds. En dat de bern hjir dus ek noch wolris wat makliker berikke kinne. Dan liket it allegear wol.
Dan liket it krekt oft binne we thús.
No dan liket it krekt oft binne jo thús. Allinne net yn Snits.
Nee net yn Snits. Net oan it kanaal.
Net oan it kanaal. Mar ik tink ek wol dat we fêststelle kinne dat dat net mear gebeure kin. Dat dat net mear gebeure sil. Jo sille net mear thúskomme.
Nee soe ik net mear thúskomme? Oh.
Dat tink ik net. Mar ik tink miskien dan al dat it dan de keunst is om it hjir sa gemakkelijk mooglik foar jo te meitsjen.
Ja dat is in keunst. Ja.
Want it liket, it liket my helemaal niks om de hiele dei mar yn bêd te lizzen en wachtsje tot dat de dea jo heljen komt.
No, de dagen binne inderdaad wol lang ja.
Dy binne wol lang hè. Ja. Ja.
En dêrom sis ik fan ja der komt net ien hè. Der komt noait ien. Nee. En dus dan bliuw ik gewoan lizzen. Ja.
Ja, dan bliuwe jo wol lizzen. Ja. Mar op sich it is wol smûk at de ferpleechkundigen even delkomme. Althans ik lês yn de rapportaazjes dat jo dat altyd wol gesellich fine.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

Ja, we hienen bêst wol wille.
Ja, toch wol wat lol. Ja, ek wol humor. Toch? Althans.

Toch? Jo hawwe, jo hawwe wol streekjes en wol grapkes.
Ja, soms wol hear, soms fyn ik dat wol grappich.
Soms fine jo dat wol grappich. Ja, ja. Mar ja goed dus wat dat betreft, hè.
Mar jo binne net mear om te sizzen dat ik aanst nei hûs ta kin of sa.

Dat kin net.
Dat tocht ik.
Nee. Dat kin net. Dat sis ik net om jo te pesten, of om jo te klieren, dêr bin ik net op út. Mar ik tink dat at jo wer nei hûs ta sille, ik lês hjir bijvoorbeeld yn jo intakegesprek dat it gas noch in kear, dat it gas oan stie, in kear.

Dat, dat, nee. Dat hawwe se fersonnen.

Ja mar iderien giet toch wol, barget toch wolris wat op 'e klean?

No ja, ik wit it ek net, mar ik fokus wol op dyn gesicht.

En it is allegear waardeloas, mar we kinne it wol in stikje minder waardeloas foar jo meitsje.

Dus wat no at wy ôfprate dat ik oan de ferpleechkundigen dêr by jo op 'e ôfdieling freegje dat sy jo moarntemoarn even ophelje foar it kofjemomint.
No. Liket my in skoan idee.
Even in kear, even in kear probearje. En at it dan niks is, dan meie jo wer op bêd lizzen gean.

En ik sil ris even belje mei dy ynnovaasjeferpleechkundige oer sa'n tablet en ik sil ris even hearre oft se noch plak hawwe by de klaverjasklup.
No. No. Ja. Ja. Dat, at jo toch sizze fan ik kin net wer nei hûs, dan moat ik der miskien noch mar it bêste fan meitsje no?

Nee. No, litte we it dan hjir mar by hâlde.
No ik fûn it moai dat jo der toch even wienen. Ha ik toch in kear besite hân.
Hawwe jo toch in kear besite hân. No dat tocht ik, ja. Ik sil wer werom nei myn kantoar. Ik sjoch jo hooplik straks wol wat faker oer de gong hinne rinnen. En oars dan kom ik hjir wer in kear del. Fijne dei fierder.